Oké. No, goeiemiddei.
Goeiemiddei.
Wêr kin ik jo mei helpe?
Ja, ik bin bliid dat ik hjir by jo bin want ik fiel my de lêste dagen al sa slop en mislik ek en ja, ik ha ek in hiel soad lêst fan diarree de lêste dagen. En no, ik kin hieltyd wol nei de wc gean. Ja, it, ik fiel my gewoan hiel min. Ik ha ek in pear kear oerjûn, ik tink tusken no en juster en no wol fiif kear. Dus ja, ik freegje my gewoan ôf fan wat is der mei my oan 'e hân? As ik it goed begryp, dan is eigentlik itgene wêr't jo it measte lêst fan ha, is eigentlik it diarree en it oerjaan?

En hoe lang, hoefolle dagen ha jo dit al?

En ja, eigentlik is dat oerjaan, dat kaam der eigentlik ek direkt by. Dus it is no toch al in pear dagen en ja, ik fiel my natuerlik allinnich mar minner dêrtroch ek. Ik probearje ek wol wat te drinken, mar ja, ik ha ek it idee dat ik dat net echt goed.
Jo hâlde it drinken eigentlik net binnen.
Nee. Nee, dat komt der ek allegear wer út en ja, ik hoech ek gjin iten sa.
Nee, dat snap ik, dat jo dan, dat jo dan net fit binne.

Nee, nee.

Ja, dêr ha ik natuerlik ek even oer neitocht. Ik tink, ha ik yts iten wat miskien ferkeard west hat? Of no ja, ik hie it idee fan net, mar ik ha wol in pear dagen lyn, ja, rauwe fisk helle en dat ek opiten. Ja, dat wie nei myn idee, hè, ik kaam gewoan fan de fiskboer en net oer datum ofsa, mar ja, miskien hat der toch yts yn sitten, ik wit it net.
Ja. Nee, dat ha jo dus en hoefolle tiid dêrnei binne de klachten kaam?
Ja, dat begûn toen eigentlik wol, ja, direkt dêrnei. Mar ja, ik ha wolris faker sayts hân, dan tinke je oan in soart fiedselfergiftiging ofsa, mar dan is dat faak ek gau wer oer en dit hâldt toch echt wol, ja, al in pear dagen oan dus ik tink ja, dat is der no ek wol út natuerlik, dy fisk.
Ja, nee, dat begryp ik. En, want ik hear jo sizzen dat jo ha foaral de diarree. Is jo dêr noch wat oan opfallen, ha jo bijvoorbeeld uh, bloed by de ûntlêsting sjoen of in protte slym?

Nee, oké. En jo hiene gjin koarts, seinen jo. Uh, hiene jo it, want it iten woe ek net, mar ha jo echt dat jo, as jo ek mar in bytsje ite, dat it fuort wer, dat it der fuort wer út komt? Of hâlde jo noch wol wat binnen?
Eigentlik wol. No ja, nee, eigentlik, ik hâld ek net in soad binnen. It komt eigentlik ek direkt wer derút.

Ja. En wenje jo allinnich?
Nee, nee. Ik wenje mei myn freon en dy, ja, dy is helemaal net siik en dy hat ek fan dy fisk iten toen, mar dy hat der helemaal gjin lêst fan.
Nee, oké. En binne jo resint noch nei it bûtenlân west hiel tafallich?
Uh, nee. Nee, dat is net resint west.
Nee, jo binne net nei it bûtenlân west.

Nee, ik hie gjin ferheging.
Oké. En, want it drinken gie net sa goed, ha jo noch it idee dat dat, hoefolle drinke jo ûngefear?
Ja, ik tink in liter ûngefear deis?

Mear krije jo der net yn. Hiene jo al besocht om bijvoorbeeld lytse bytsjes ek te drinken?
Ja, dat besykje ik, mar ja, ik krij dan hieltyd sa'n lêst fan 'e mage, dus no ja, it sjit net op. Ik ha dus ek it idee dat ik it ek net fêsthâld.

Ja, graach, ja.
No, dan gean ik earst even lústerjen. En dan gean ik even yn jo búk, gean ik even, gean ik der even oerhinne tikjen, as it ergens pynlik is, moatte jo it even oanjaan.
Ja, dit docht ek direkt wer sear.
Alles docht sear eigentlik oeral.
Ja, eigentlik de hiele búk.
Ja.
Ja, docht allegear.
Oké. En as ik deryn druk, is it bepaalde stikken noch pynlik of is it op?
Ja, nee, dat docht ek sear hear, as jo der sa op drukke.

Ja, en foaral dêr.
Ja, oké. No, hielendal goed. Dan tink ik dat jo in, ja, eigentlik gewoan in, toch wol yts fan in ynfeksje ha.
It is toch net yts fan term, ja, termkanker? Ja, myn heit is dêr ek oan stoarn, en hè, dit docht my dêr wol hiel erch oan tinken, dizze symptoamen. Dus ja, ik sit wol wat yn 'e stress, fan soe it dat dan wêze? No sizze jo, it is in ynfeksje, mar wiist dat dêr dan ek op?
Ja, dit, ja, wat jo no ha, wiist eigentlik foaral op in ynfeksje, hielendal omdat jo no, ja, omdat it eigentlik ynienen ûntstien is. Wat je sjogge mei darmkanker, is dat it eigentlik wat, ja, toch wat geleidelijker ûntstiet. Uh, want binne jo resint noch in protte ôffallen bijvoorbeeld?
Uh, nee, dat falt wol wat ta.
Nee. No, wat je dus faak sjogge by darmkanker, is dat minsken ek, ja, op in gegeven momint in protte, ek echt in protte ôffallen geane en dat it eigentlik dus net sa, ja, dat it net sa akkút opkomt.

Nee, en ja, de diarree dy't jo, de diarree dy't jo ha is eigentlik foaral ja, wierskynlik is it in firus dy't jo, no, wêr't jo mei yn oanrekking west ha en dy prikkelet no eigentlik jo, ja, jo darm hiel bot.

Dus fandêr dat jo ek, as jo, ja, as jo wat ite, dan krijt, dan fielt jo mage dat yn prinsipe en dan kin it dus bêst wol wêze dat jo mislik wurde en kin it ek wol wêze dat jo dan wer in soart fleach mei diarree krije.

En is dat dan kommen troch dy rauwe fisk?

It kin ek ergens oars troch komme.
Ja, it kin ek sa in firus wêze, wat jo, ja, wol faak sjogge, is dat it inderdaad, wat jo sels al, ek al seine, fan as it in normale fiedselfergiftiging is, faak ha jo dan nei twa dagen dat it eigentlik wol wer, dat it wol wer opknapt. Uh, en dit, ja, dit spilet yts langer, dus ik fermoed dat dit gewoan in firus is.
En is it net yts fan, jo sizze in ynfeksje, mar yts fan in wjirm ofsa, wjirmen? Dat kin toch ek dit effekt hawwe, of?
Ja, wat jo dan, wat jo dan ek faak sjogge is dat jo it of, ja, dat jo it ofwol sjogge, ek dat jo it yn 'e ûntlêsting wol sjogge en ek dan soe it net, ja, is it faak net sa akkút dat jo sizze fan hé, ik ha no ynienen in protte, der in protte lêst fan.

En ek dan soene jo wol ferwachtsje dat jo in protte ôffalle soene.
Ja, oké.
En dat, ja, dat sjogge we eigentlik net. Dus op dit momint is it eigentlik sa akkút dat we sizze fan ja, it meast wierskynlike is dat it no, ja, toch in maagdarmynfeksje.
Ja. Dus dat is eigentlik net sa slim, of binne dat wol slimme ynfeksjes?
Nee, dat is eigentlik net, dat is eigentlik net slim. Wat jo, ja, wat jo sjogge, is dat dat faak binnen in wike of twa wiken eigentlik wol, faak wol wer better giet.
Ja. Kin ik dêr dan ek medisinen foar krije?

Ja, dat hat eigentlik bewezen net sa'n hiele, net sa'n hiel folle effekt. Uh, en ja, ek foar de diarree soene we eventueel yts foarskriuwe kinne, mar dogge we eigentlik ek leaver net.
Nee, gjin diarreeremmers?
Nee, wat jo dan sjogge is dat dy ynfeksje, dy't jo lichem probearret út te heljen, dat dy der eigentlik langer yn sitten bliuwt. Uh, ja, dêr wurdt it eigentlik allinnich mar slimmer fan.
Ja.
Dus it is puer, witst, wy snappe natuerlik dat diarree hiel ferfelend is, hielendal as je ergens wêze moatte of ja, as je ergens hinne moatte. Dus yn dy gefallen wolle we it noch wolris foarskriuwe. Uh, mar foar de rêst, ja, dogge we it eigentlik leaver net, tenzij oft jo dus, ja, of dat it echt hiel ferfelend is, of dat jo echt útdrûgje.

Uh, dus it is foaral belangryk dat jo yn dit gefal foaral genôch drinken bliuwe, ek eigentlik ekstra drinke.
Ja? Want ik ha dus it idee dat ik dat net goed fêsthâld, dat focht.
Nee, dus ja, it advys dat we dan jouwe, is dat jo echt faker lytse bytsjes dogge. Wat je ek sjogge is dat faak, mei bijvoorbeeld lij wetter, dat dat prettiger is foar de mage ek. Dus dat jo sizze fan hé, ik doch bijvoorbeeld elke fiif of tsien minuten doch ik even ien of twa slokjes en dan passearret dat eigentlik hiel snel en dan kinne jo toch dêrtroch probearje om safolle mooglik focht eigentlik deryn te krijen.

Uh, ja. As dat no echt net slagget, dan ja, nim dan even kontakt op. Jo soene ek eventueel ORS helje kinne, dat brûke we noch wolris. Ik wit net oft jo dat kenne?
Ja. Ja.
Dat soene jo ek brûke kinne mar ja, dat, yn prinsipe probearje we it earst gewoan mei normale, ja, gewoan normaal wetter.

Nee, oké.
Dat, ja, dat falt. Nee, dat falt mei.

Dat is net, foar in pear dagen is dat net slim. Jo meie ek gewoan probearje om yts lichts te iten of ja, ja, dat jo it gewoan probearje, safier oft it giet. En as it net giet, is dat ek goed.
Ja, oké. No ja, ik tink dat ik dan, foar no bin ik wol reedlik gerêststeld. Ik, ja, ik tocht earst noch fan miskien wize jo my wol troch nei it sikehûs foar in ûndersyk, mar.
Faak dogge we dat yn earste ynstânsje net, dus dan, ik probearje it no earst even, wy sjogge it earst noch even oan. Mocht it no echt hiel lang trochsette, dan moatte we der noch even fierder yn foarsjen.

En ek as jo bijvoorbeeld hege koarts krije of no ja, dat soarte dingen, lit it ús dan even witte, dan wol ik jo noch wol graach even wer weromsjen.
Oké. No, dan wit ik foar no wol genôch tink ik.
Goed, dan dogge we it sa.
Ja. Dankewol.